No, goeiemiddei.

Ja, no, ik bin eigentlik wol in boekleafhawwer en dan bin ik no ek oan it lêzen, mar ik merk dat ik it net mear helemaal kin, foar elkoar krij om de letters te sjen, mar as ik it boek dan wat fierder hâld, dan wol it wol, mar nei in tiidsje, dan krij ik ek alwer pineholle, dus dêr hâld ik ek mar wer mei op.
Oh, wat skande. Dat is ferfelend. En it is dus allinnich it sjen wêr't jo lêst fan ha? It lêzen bedoel ik.
Ja, no ja, mei it lêzen, mar gewoan, as yts tichtby my stiet, dan kin ik it net sa goed sjen, dat is in bytzje wazich. En wat fierder ôf, dan wol it wol wer, mar tichtby net.

Nee, nee. En as jo uh, sa sjogge, sjogge jo dan ek grimeltsjes foarby kommen?
Nee, ha ik gjin lêst fan.

Uh, no, ik, as ik nei jo sjoch, dan sjoch ik it gesicht noch wol in bytsje, mar dêromhinne is wol wat.

Ja, net skerp.
Net helemaal skerp.
Nee. En jo hienen hielendal gjin bril?
Nee, ik ha ek noait in bril hân, mar ik ha der ek noait lêst fan hân earder. Dit is foar it earst dat ik tink fan no, ik sjoch it net sa goed mear.
Nee. Oké. En binne jo ek nei in optisien west of yts dergelijks?

Ja, kloppet. Uh, en even tinke hear, uh.
Soe ik no in bril moatte?
As ik it sa hear hè, it kin ek staar wêze wêr't jo lêst fan hawwe, of it kin, of it kin inderdaad wêze dat jo oan 'e bril moatte. Mar dan soe ik jo even trochferwize moatte.

Staar, ja, dan wurdt de lins op in gegeven momint wat troebel, en it kin bêst wêze dat dat no de oarsaak is wêrtroch't jo net mear sa goed sjen kinne, mar it kin ek wêze dat jo eagen minder wurde en dat jo straks gewoan oan in bril moatte. Dus ik tink dat it goed is dat we jo even trochmjitte litte kwa eagen.
Ik kin der net sels noch wat oan feroarje?
Ik soe toch earst even nei de optisien gean om te sjen fan goh, uh, hoe is it mei de sterkte, hè? En uh, en sy kinne sjen fan no, dit liket mear op staar, dan krijst wer in trochferwizing nei de, nei it sikehûs, foar in eacharts.
Dus dan moat ik even in ôfspraak by de optisien meitsje.
Ja, want as ik it sa hear, is it no net in akkút probleem, hè, jo ha gjin pine. Uh, jo sjogge gjin grimeltsjes, jo sjogge gjin flekken foar de eagen, dus kinne jo it inderdaad even ôfwachtsje mei, mei de optisien.
Dan sil ik dêr even hearre.
No, dat is goed.
Bedankt. Dit is hiel koart.
Dit is inderdaad hiel koart.